Ja, ja, ik bin Jan Dykstra, ik kom hjir foar myn frou eigentlik. Dy is, ja, dy is bêst wol, ja, min, min ter been, sizze se dan. Dus har fuotten dy dogge it net sa goed, se hat it foaral yn 'e ankel en it is hiel sneu foar har en ik kin der muoilik oerwei eigentlik, want ik wol har hiel goed helpe mar ik merk dat it, ja, dat se steeds minder oan my hat. Dat fyn ik hiel lêstich eigentlik, fandêr dat ik hjir toch even delkom. Ik begriep dat jo hjir dêr, of mei ik wol dookje? Wat wolle jo dat ik sis?
Ja, jo meie wol do sizze hear.
Ja, oké, ja. It hinget der in bytsje fan ôf moat ik earlik sizze, ja, dus bedankt datst my helpe wolst yn ieder gefal, want ik bin der wol in bytsje, bytsje, no ja, bytsje fan ôf.

No, it iennige, nee, dat is net it iennige nee. Der binne wol noch wat mear dingen, mar dat is foaral de lêste, lêste wike, is it dy ankel echt opspile sis mar.
En hoe kin dat?
Ja, se hie altyd wol wat lêst fan 'e rêch ek. En uh, ja, it is gewoan hiel lêstich, dat wie folgens my iets fan, mei de, dokter hie lêsten ek al sein dat it yts mei de botten, yts mei oste, oste, no yn ieder gefal, de botten wiene net sa sterk mear. Út. is se net mear folle derút west, mar we wenje moai oan 'e bosk dêr, by riis, mar dat, se komt der eigentlik net mear út. dat fyn ik hartstikke sneu, it is hartstikke moai waar no de lêste skoften, mar dat wol net sa goed en dan, dan hâldt se it net en dan, ja, dan sjit it der gau by yn, dat se ek net har bêd út komme moat.
En no ja, hè, ik hear dat, dat jo ek dus by de húsarts west binne, dy hat dan tink ik sein dat jo frou osteoporoaze hat. Uh, hè, dat, no ja.
Ja, dat wie it, ja.
Ja. De botten wurde, hè, hoe âlder oft de minsk wurdt, de botten wurde minder sterk en op in gegeven momint dan kin dat sliten gean no ja, en dan op in gegeven momint, as dat sa hurd giet, dan prate je oer osteoporoaze. Uh, dus hè, dat betsjut dat dyn botten steeds brosser wurde en dat kin der bijvoorbeeld foar soargje dat inderdaad, dat gewrichten folle sneller sear dwaan gean. Dus bijvoorbeeld, hè, de rêch is bêst wol in grut gewricht, in ankel is ek wol in gewricht dat in soad brûkt wurdt, dus hè, dat binne wol dan op in gegeven momint dingen wêr't lju mei osteoporoaze wat mear lêst fan krije kinne. Wat, wêr helpe jo har no op it stuit mei op in dei?
Op in dei, ja, dêr, dêr fregest my wat. My wat. ja, it begjint natuerlik moarns al, dan moat se noch út bêd komme en ja, ik tink fan ja, ik lit har moai eventsjes, even, even in oerke of twa, toch even langer noch even. Want ik fyn it wol hiel sneu altyd dat se sa'n pine hat. en dan, ja, dan help ik har eigentlik al mei it moarnsiten natuerlik. se moat even wat ontbijte en dan, ja, dan meitsje ik dat even wat iten. Stikje bôle mei tsiis. No, dan úteinlik, ja, út bêd komme, mei de ankel, of ankel, mei de rêch, dat giet toch wol hiel dreech, dus dan help ik har sa goed as ik kin natuerlik wol even út bêd. En dan uh, ja, dat se dan úteinlik, ja, by de tafel komme kin.
Ja, dus hè, jo helpe har dan moarns even mei it út bêd kommen. En ek mei it oanklaaien dan?

No, dat giet, dat wol se wol, mar dat slagget eigentlik net.

Nee. Dus dan hâlde jo har oan 'e earm tink ik dan altyd?
Ja, ja, sa goed as ik kin.
Ja. No, dan giet se oan tafel sitten en jo hawwe dan it ontbijt al klear. Kin se sels noch ite? Kin sy mei de hannen bôle of har leppel foar de Brinta beetpakke en dan sels ite? Of?
No, dat slagget wol, mar ik merk dat it de lêste skoften wol wat minder, of wat dreger wurdt. Dat is dan dat, ja, dat lit ik har no wol dwaan. Ja, ik hoopje dat it noch wat bliuwt
Ja. No goed, en dan is se klear mei iten en dan, oh ja, dêr tuskentroch. Waskjen en dûsen, docht se dat noch sels of helpe jo dan?
Ja, dan help ik wol, ja.
Ja, oké. En it toskepoetsen?
Toskepoetsen, uh, ja, dat, ja, om 'e dei. Soms wol, soms net, dat ik help. Soms slagget it wol, mar ja.
Oké, oké. En as se nei de wc ta moat? It op 'e wc setten, it fan 'e wc ôf, it harsels wat skjinmeitsjen? Slagget dat noch?
Ja, dat slagget sa goed as mooglik noch krekt, ja.
Oké, oké. It liket my bêst wol swier foar jo, want hoe't ik it hear, ha jo eigentlik in hiele dagtaak deroan en dat is fansels net slim, it is jo partner en dêr hâlde jo fan, mar it liket my wol hiel swier foar jo.
Ja, dat is it úteinlik wol, ja. Ja, ja.
Want hawwe jo noch tiid foar josels?
Nee, watst seist, it is wol echt in deitaak, ja. Dêr komst eigentlik net oan, oan ta, dat wol hast net, nee. Uteinliks is it ek mei, ja, dat binne faak mominten dat se even wat help nedich hat, dus der binne ek net lange skoften datst even wat foar dysels dwaan kinst. Soms sit ik even mei de krante by de bank of even foar de telefyzje. Telefyzje, mar ja, tsien minútsjes en dan is it toch ek wol even gewoan, dan se even wer opstiet of even wer wat drinken krijt. No ja, dat is net folle tiid.
Nee, nee. Dus uh, as ik it sa hear, behalve krante lêze en miskien in blokje troch de tún as jo dy hawwe, mar foar de rêst is der net in hiel soad romte.
Nee, fierder net.
Nee. En hawwe jo sels ek hobby's?
Uh, ja, ik soe hast sizze, dat hie ik wol. Dêr kom ik no net sa goed oan ta natuerlik. Ik mocht wol graach even troch de bosk kuierje, dat die ik altyd hiel graach. Ja, noch steeds wol, mar dat wurdt, sa no en dan as de bern, ien fan de twa, no ja, we ha trije, mar dy't yn 'e buert binne, yn 'e buert wenje, as dy delkomme, dan gean ik noch wolris ien kear yn 'e, no, wat is it, ien kear yn 'e moanne, ien kear yn 'e twa wiken miskien, dat ik toch even, toch der even útgean. Ja. Ja, ja. Dan wol even in kuierke, dan bin ik even in healoerke even fuort.
Ja, dan binne je even in healoere even fuort, ja. Ja, dus ien kear yn 'e twa wike ha jo even in healoere dat je tinke, no.
Ja, ja, soms in kear net natuerlik.
Nee, nee. En jo ha twa bern sizze jo?
Nee, trije, trije.
No, trije, twa wenje tichtby. Oké. En hawwe de bern troch hoe't it thús rint?
Ja, no ja, wol in bytsje natuerlik, mar ik fertel it measte net, nee.

No, ja, wolris, mar net te lang. Nee, nee. Gewoan even.
En wêrom wolle jo it der dan leaver net oer ha mei de bern?
No ja, ik merk dat se hiel erch drok binne, dus dan fyn ik it noch wolris lêstich om dêr, ja, dêr wolst ek net tusken komme.

Nee, se hawwe ek in baan, en ien wurket ek noch op sneon noch wolris en dan, ja, dan wol it oars even net.
Mar hawwe de bern sels ek noch bern?
Uh, no, de iene wol, fan dy twa bedoel ik, en dy tredde dus ek, ja.

Ja, ja. Mar ik bedoel even om oan te jaan wa't dy de tiid ha natuerlik, ja. Degene sûnder bern, dy is wol echt hiel drok beuzich, dy wurket eigentlik wol seis dagen yn 'e wike. Dan ha ik it soms it idee, echt wol drok, ja.

Ja, wolris, wolris. Ja, dat is, ja, we wenje wat oan 'e lange dyk, net yn in doarp sels, mar wat bûtenom. En de buorlju dy binne inderdaad net hiel fier, mar toch wol eventsjes, stiest net samar foar de doar, foar ús gefoel dan net, hè. Ast sa âld bist as my, dan hast dat toch wol wat. Dan is dat wol wat in ôfstân, ja.

Nee, ja, rinst wolris by se del, bijvoorbeeld, ja, ja. It wurdt net in lang gesprek.
Nee, nee. Nee, oké, goed. Dus as ik it goed begryp, hè, jo pakke no dus it grutste diel fan de mantelsoarchtaken, want dat binne jo no, jo binne mantelsoarger.
Ja, sa hjit dat, ja.
Ja, dus jo pakke it grutste diel fan 'e mantelsoarchtaken op. Uh, jo hawwe twa, trije bern, wêrfan twa tichterby wenje, mar eigentlik ha de bern it bêst wol hiel drok fine jo.

En dus belêste jo se fierder ek leaver net mei wat der thús allegear spilet.

Jo ha wol wat buorlju en wat freonen, mar dat wennet allegear krekt wat fierder fuort.

Mei de buorlju ha jo miskien net sa'n hiel soad kontakt.
Nee, komst der ek net safolle oan ta.

En uh, om noch even fierder te gean op jo taken. Want hè, it itensieden bijvoorbeeld, siede jo noch sels iten?
Ja, ja, dat wol, mar it slagget net altyd. Ik bin sa drok úteinlik, dat ik probearje wol de measte skoften, mar faak ien kear yn 'e wike dat it echt, echt goed slagget. In simpele maaltyd dan, fan ierdappels

Hoe moat ik it foar my sjen?
Ien kear yn 'e safolle tiid, dan komme de bern ek wol even del, dan helpe dy der wol even mei en ja, faak, faak probearje je toch even, even wat te bestellen soms toch noch wol even, ja. As it tafallich wat wol, as er wat iepen is, dan, ja, op dy manier wat inderdaad. En dan soms ek wol in salade as dat myn frou better falt op 'e, op in hite dei bijvoorbeeld.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
Ja. Ja, oké, dat is dúdlik. En uh, no, ha ik noch in pear fragen. Boadskippen, ik nim oan dat jo dy dan sels ek noch dogge?
Nee, nee, de boadskippen, dat slagget my net, nee.

Oh, no dat is hiel tûk fan jo, ja.
Ja, ja. Ik probearje se fierder ek net te belêsten natuerlik, mar ja.
Nee, mar op sich, ja.
Ja, nee, oars slagget dat net.
Dat is tûk, nee.
net te dwaan sa, nee.
En uh, even neitinke, uh, de finânsjes? Dogge jo dat sels ek noch?
Ja, dêr kom ik eigentlik meastal net oan ta.

Nee, as it gebeure moat, dan doch ik it wol sels, ja.
Mar der komt in rekken op 'e matte fan, fan, nim ris wat, de Ljouwerter courant, dan betelje jo dy sels? Of ha jo dan miskien ien fan 'e bern dy't it docht?
Uh, dy betelje ik noch wol sels, ja.

Ja, ja. Dan, as it echt net wol, dan in inkeld dinkje, sa as de Ljouwerter krante sels bijvoorbeeld, dy ha ik dan wol oan myn bern frege, want dat betelje we wol. Mar it measte probearje ik toch noch wol sels, ja.
Oké, oké. En hoe fiele jo josels, sis mar, hoe fiele jo je de lêste tiid? Binne je
Eigentlik wol hiel drok, ja, ja, it is hiel sneu foar har dat se dan sa, ja, safolle help, ja, it klinkt sa sneu, mar dat se safolle help nedich hat. Mar ja, bist der toch wol in soad mei beuzich ek ja. Sa sneu dat it sa giet mei har.
Ja. Want se hat no foaral lêst, hè, fan wat ik hear, fan osteoporoaze. En fierder? Heart se fierders alles noch? Sjocht se fierders alles noch?
Uh, sjoch, mei in lêsbril giet it noch faak wat wol reedlik, of in bril, mar dy ferjit se wolris. Mar uh, en fierder, ja, hearre. Ja, reedlik. Ytsje lûder prate soms, mar it giet op sich noch wol.
Ja, dat giet op sich noch wol, oké, dúdlik. No ja, dan hear ik bêst wol in hiele, wat ik sakrekt ek al sei, bêst in hiele swiere dagtaak foar jo.

Want wêr hiene jo help mei wollen?
Uh, ja, ik moat wat struktuer, strukturele help, want ik bin sels al, no ja, ik besjoch it per dei eigentlik, ik soe wol graach wolle dat der wat rêst yn komt yn feite. Ik wol wol graach ek wer even sjen dat, no, dat ik der net oeryn sitte hoech as ik moarns it moarnsiten klear ha of it jûnsiten noch komt bijvoorbeeld. Dat der struktureel oanpakt wurde kin, want dat is, no ja, wat ûndersteuning.

Ja. No ja, goed, ik ha sels natuerlik ek even kontakt hân mei de thússoarchorganisaasje by jo yn 'e buert.

En no ja, wêr't sy help mei biede kinne, is help mei waskjen en oanklaaien.

En dan geane se jo frou út bêd helpen. No, en dan helpe se har mei waskjen, mei oanklaaien uh, eventuele medisinen klearsette as dat nedich is.
Ja, presys.

Ja, sorry, wie dat no yts mei iten noch derby? Ik wie der even uh.
It iten, dat is krekt wat in oare saak. Want hè, jo frou falt sa't it no liket gewoan ûnder de soarchfersekeringswet en ûnder de soarchfersekeringswet mei thússoarch gjin iten klearmeitsje.

Dat is dan hjoed-de-dei sa, hè.
Ja. Stel, jo frou mocht no noch mear achterút gean, en hè, jo sizze, ik kin dat echt net mear oan. Dan kin de thússoarch foar jo frou in oanfraach dwaan op in WLZ-yndikaasje.
In WLZ?
Wet langdurige zorg. WLZ-yndikaasje. No, en dan op basis fan dy yndikaasje, as sy dy krijt, want de thússoarch moat dan bewiis oanleverje. Wêrom fertsjinnet ien in WLZ-yndikaasje? Uh, op basis fan dy yndikaasje mei de thússoarch, mei dan wol iten klearsette.

Sjoch, uh, jo relaasje mei jo frou, sa't dy wie, dat sil net hielendal mear sa as normaal wurde, want jo binne de iennige dy't fjouwerentweintich sân by har ynwennet. Dus hè, dy hele mantelsoarchrol, der is in kâns dat wy dat helemaal foar jo fuortnimme kinne.
Nee, dat bliuwt toch noch wol.
Ja. Mar it soe miskien al wol folle nofliker wêze as jo frou help krije kin mei it waskjen en mei it oanklaaien, mei de medisinen, dat dy klearset wurde. Miskien dat, no ja, dat de thússoarch, of de wykferpleechkundige jo ek helpe kin mei it oanskaffen fan middelen sa as in rollator of in stok.
Oh ja. Ja, dan soe se sels noch in eintsje.
No ja, bijvoorbeeld. Want sa't ik it no begryp, hat jo frou net in rollator.
Nee, nee, dêr binne we noch net oan takommen, nee.
Nee, nee. Mar as je net witte wêr't je it sykje moatte, dan is dat natuerlik bêst wol in taak. Fia de wet WMO, fia de gemeente, kinne je bijvoorbeeld in, no, ek in scootmobyl, mar ek soksoart dingen as in rollator of dat soart guod, dat kinne je wol oanskaffe litte.

En faaks wurdt dat ek noch wol fergoede troch de soarchfersekering, as jo sjen litte kinne dat jo frou dat echt nedich hat.

No, goed. Dat is dan alwer in steun mei it rinnen bijvoorbeeld, dan hoege jo har net mear te helpen mei rinnen.
Net mei rinnen, nee.

No, en in hiele simpele fraach. Watfoar stuollen hawwe jo yn 'e wenkeamer?
Watfoar stuollen? Ja, no ja, gewoan.

Ja, gewoan normale stuollen yn 'e wenkeamer.

Mar we ha in pear maklike stuollen wol, dy binne noch fan myn heit west, ja. Ja, dy stean der ek wol in skoftke, mar dy binne wol moai.
Ja, binne moaie stuollen.
Moaie, moaie brune stuollen. Echt lear, bijvoorbeeld. Fierder noch in pear stuollen, mar ús ytkeamer en ús wenkeamer sitte oan elkoar, dus dan ha we soms de ytstuollen, ien bank, dy brune stoel en dus de stuollen dy't we yn 'e ytkeamer ha.

Oh, dy gean wat omheech.
En dy kiperje in bytsje, want no moat jo frou wierskynlik fanút de djipte fan har stoel omheech komme. En as se dan al sa'n lêst hat fan 'e ankel en fan 'e rêch, kin se úteinlik ek lêst krije fan 'e pols.

En, no, it hjit in sta op-stoel, ik soe der ris even, it is, nei alle earlikheid, it is net in hiel sjarmant gefal.

De stoel kin har dêrmei helpe.
Ja, ja. Moat ik dat dan sels noch sykje?
Ja, faaks, jo soene even ien fan 'e bern freegje kinne.

Om dêr mei jo om út te sjen, want no, dat is wol tink ik yts fan advys wat ik jo meijaan wol. Ik soe dit no toch mar wol even mei de bern beprate, dat it net goed giet mei jo mem, of mei jo partner, mei hun mem. Want uh, hè, jim wurde alle twa aanst, jim wurde gewoan âlder.

En osteoporoaze wurdt net better.
Oh, nee, dat is ek sa.
En hè, de kâns dat jo frou aanst fallen giet, as se dat net al docht, is wol grutter. Uh, ik wol jo net bang prate.
Nee, nee, dat moatte we net ha natuerlik.
Mar dat heart der wol, dat is wol in risiko. En dan hearre, hè, dan fertsjinje de bern it ek om te witten hoe't it thús giet. Hè, want jim binne wol hun âlders.
Ja, dat is ek wol sa, ja.
En dat is wol in hiel muoilik ûnderwerp om oan te snijen, dat snap ik.

Want uh, wat ik sis, as jo frou wol in kear ferkeard terjochte komt en dy brekt wat en de bern sizze no ja, hoe kin it no dat mem yn ien kear fallen is? En dat soarte dingen, hoe moatte je it dan útlizze? Dat is natuerlik, dat is.
Nee, nee, nee. Nee, dat is gjin, nee, nee, dan is it better, ja. Nee, dan is it better. Ja, dat moat ek net.
Want falt jo frou?
Ik ha it idee dat dat net sa gebeurt, mar it streamt my in bytsje oer. Ik kin no net mear, folgens my is it wol in kear gebeurd, mar ik wit net mear presys wannear.

Nee, mar ja, ien of miskien twa kear.
Ien of miskien twa kear.

En krije jo har, krije jo har dan sels omheech?

Ja, dy, ja, nee, mar dat tocht ik ek, ja, no ja, oare deis even, wat wie it no? Ja, deselde dei noch, toen binne we noch wol even by de húsarts west, ja, mar uh, ja, dy, op dy manier is it toen wol slagge.
En wie dat noch foar de osteoporoaze? Of hie se toen de diagnoaze al?
Nee, ja, dat wie rûn dy tiid hinne. Ik wit net mear presys hoe as wat. Nee, ja, of derfoar of dernei, dat wit ik sa even net mear.
Ja, oké. En hè, ien kear wie jo dochter der dus by. En de oare kear, toen wiene jo wol allinnich?
No, ik wit eigentlik net mear oft dat toen, oft dat dan deselde kear wie, ik sit even nei te tinken, ja miskien. Ja, folgens my haw ik toen drekst de húsarts, folgens my wie ik toen wol allinnich, ik wit it even net mear helemaal helder.

Ja, it is ek hiel folle, ja.
Ja, ja.
Ja, dat snap ik.
Mar toen de húsarts, ja, toen wie it noch wat earder op 'e dei, toen hie de húsarts. Toen kaam dy even del, ja, dat wie it ek, ja. Dat wie it ek, ja.

Ja, dat, jo kinne gewoan by de wykferpleechkundige freegje fan goh, ik soe in alarmearring oanfreegje wolle foar myn frou en uh, no, dat leit de wykferpleechkundige leit wol fierder út hoe't dat presys, it oanfreegjen an sich yn syn wurk giet. Mar dan wurdt der dus in alarm oanskaft foar jo frou en dan wurdt in kastje oansluten en uh, stel, jo frou komt no nachts, nei de, se moat nei de wc ta, en se komt nachts te fallen. Hoopje natuerlik net dat dat gebeurt, mar stel.
Nee, dat se my net om wekker makket.
Nee, nee.
Nee, oh ja, dat se dan sels.
Ja, no ja, goed, sy moat nei de wc. No ja, se glydt út of se strûkelt en se leit op 'e grûn en jo hearre it net, dat kin gebeure. No, dan kin sy op dy knop drukke, dan giet der in sinjaal ôf of in, ja, dan giet der in sinjaal ôf nei de alarmsintrale, dy is fjouwerentweintich sân berikber. En dy bellet dan earst fia it kastje, goh, mefrou, wêr lizze jo? En eigentlik skeakelje se dan altyd, hè, stel, it is per ûngelok, dan kinne je dat fia dat kastje ek even hearre. Mar stel, jo frou dy seit no, ik lis op 'e grûn, ik kom net mear oerein, dan kinne se de nachttsjinst fan de wykferpleging belje. Dy komt dan binnen om jo frou oerein te helpen en fierder even te sjen hoe't it mei har is en oft se.
Ja dat soe wol, wol better wêze, ja. Dat is it bêste ja.
Ja, no, presys. Mar dan is dat miskien wol even yts wat jo meinimme kinne nei it, hè, nei de wykferpleging ta. Of wat ik even foar jo beprate kin mei hun.

No, even tinke. No, sy soe dan, hè, dêr ek help mei krije kinne. En even in gekke fraach, mar wat docht jo frou eigentlik foar harsels op in dei?
Foar harsels?
Ja, hat se sels noch hobby's?

Ja, ja, dêr hat se echt nocht oan. Ik wit net mear hoe't dy romans hjitte, mar fan dy Ingelske skriuwer. Ach, ik wit it net mear.
No ja, dat makket ek neat.
Nee, mar dêr hat se hiel folle, ja, dêr hat se wol nocht oan.

Oh ja, ja. Ja, presys, dat woe ik ek noch freegje, dagbesteding, ja. Want dan soe ik sels natuerlik ek wer even in kuierke meitsje kinne of even, even by de buorlju op besite ofsa.
Ja, of even nei in bern dat wat fierder fuort wennet, dêr even nei ta.
Ja, ja. Presys, ja. De bernsbern. Ja.
Ja, inderdaad. No ja, goed, hè, en dat is faaks wol even in stap foar de partner, om dêroan ta te jaan. Want minsken skrikke wat ôf as je sizze, no, jo gean nei it fersoargingstehûs ta foar dagbesteding. Dan binne der in hiel soad partners en dy begjinne dan te steigerjen fan dêr wol ik net nei ta. Mar se ha hiele, hè, want ik ha it idee dat jo frou kognityf, yn 'e holle, noch wol goed is.

Oh, troch in taksy?

Wurdt moarns ophelle troch de taksy en dan middei, dan krijt se dêr in bakje kofje en dan dogge se dêr in spultsje mei pingpong of sjoele of no, inderdaad lêze, puzelje of sels in blokje om, dogge se ek noch wolris as it moai waar is. No, se krijt har middeisiten en dan om in oer of fjouwer, dan wurdt sy wer thúsbrocht.
Oh ja. En is dat dan ek djoer?
No, dat kinne jo inderdaad ek wer oanfreegje fia de wet WMO. Dus dan soene jo even.

WMO, ja. Dan moatte jo even yn petear gean mei de gemeente. Faaks is der wol in oandachtsfunksjonaris of ien dêr't je.
Dus je ha dus WLC en WMO.
We had de WLZ mar dat is foar jo noch net fan, no, noch net fan tapassing. Dat is, stel, jo frou soe echt hiel hurd achterútgean. En se moat nei it fersoargingstehûs ta.

Want dat kin natuerlik ek gebeure, hè.
Dat is foar letter dus.
Dat is foar letter. We probearje no earst gewoan even wat rûn te breien mei eventuele, no, gewoan fia de soarchfersekeringswet, dus dat soe dan betsjutte dat hè, dat moarns en jûns thússoarch komt, dat jo frou nei de dagbesteding giet.

En it skjinmeitsjen?
Ja, sa goed mooglik hear. Ja, sa goed mooglik, dan doch ik it it leafst noch even sels, ja.

Ja, no ja, jo kinne dêr help by krije.
Ja, ja, dat kin natuerlik wol ja. Ja, ja. De bern bedoelst, of?
No, no, de húshâldlike help dat is dan hè, ien dy't ek even fanút de WMO ynset wurde kin en dy komt dan gewoan ien kear yn 'e wike foar twa oerkes del om even in doekje oer it dressoir hinne te heljen of even om in waskje oan te setten.

Ja, dat kinne sy dan dwaan. No ja, dus hè, dat binne al trije dingen. Dat soe dan de thússoarch wêze, dat soe dan dagbesteding wêze en dat soe dan húshâldlike, hè, skjinmaak wêze kinne.
Oh ja, dat binne trije, ja.
Dat binne al trije dingen. No, de wykferpleging, dat, hè, dêr ferbyn ik jo aanst mei, dan help ik jo dêr ek fierder mei. En dy twa dingen fia de gemeente, dus húshâldlike help en dagbesteding, sels dat soe de thússoarch noch wol foar jo regelje kinne. Hè, se nimme jo dan wol mei yn it petear, mar hè, as jo tinke, dat is my in fierstente grutte wirwar fan allegear konneksjes, dan kin de thússoarch dat ek noch oppakke. No ja, mei helpe. Mar stel, hè, jo wurde aanst allegear âlder en stel, it giet aanst in stik minder goed thús, jo frou hat echt konstant soarch nedich, dan soe der in WLZ-yndikaasje, dat docht ek de thússoarch, hoege jo niks oan te dwaan, dy kinne dan in yndikaasje oanfreegje. Uh, en no, dan kin it wêze dat jo frou nei in fersoargingstehûs moat.

Mar dêr sit noch in hiel soad stappen oan foarôf.
Wat stappen tusken, ja.
Ja, mar ik soe wol.
Ja, we ha natuerlik it leafste, ja.
It leafste gewoan thúswenjen bliuwe, mar ja, goed.
Ja, dat seit sy ek altyd, ja.
Ja. Ja, dat snap ik, ja. Mar in fersoargingstehûs is net it ein fan 'e wrâld, it is net, it is net it alderslimste wat der gebeure kin. En stel, de thússituaasje is net mear langer hâldber, hè, jo frou hat fjouwerentweintich sân soarch nedich. Dat is, dan triuwt it.
Dan komt it dêr wol op del inderdaad, ja.
No, straks komt it dêr al op del en fjouwerentweintich sân soarch, ja, dat kin de thússoarch ek net biede en dat kinne jo ek net biede. Dus goed, hè, ik, hè, ik wol jo net bangprate, we binne der ek noch net oan ta, oan in opname, mar dat is miskien al yts wat je, of wat de wykferpleging wol mei jo frou bepraten giet.

No, dat is wol, ja, in skoft lyn is it wol in bytsje foarbykommen, mar eigentlik ha we it der net sa oer hân en ja, fyn it altyd sa, ik wol der leaver net oan tinke, nee.

Nee, nee. Se kin noch bêst wol, ja, goed sokke ûnderwerpen kin ik net goed oer.

Ja, dêr kin ik net goed oer.
Nee. No, dat is miskien wol yts dan ek foar de wykferpleging, om it dêr mei jo frou oer te hawwen. Hè, wat har miening dêroer is. Want it kin bijvoorbeeld wol sa wêze dat jo frou seit no, as it echt, as it libben mear lijen wurdt, hè, dan wol ik net mear.
Ja, as der gjin útsicht oan is, ja.
No, mar dat is yts dat de wykferpleging fansels wol mei jo frou bepraat.

Ja. Ja, dat is ek wol oan har úteinlik.
Ja, úteinlik al, ja.
Ja, ja.
Ja. Mar it makket it net in minder pynlik ûnderwerp fansels.

Nee, nee. Dus goed. No ja, hè, wat we no dus bepraat hawwe, is ik sil even belje mei de wykferpleechkundige, of mei de thússoarchorganisaasje, dat jo dus twa kear deis thússoarch ha wolle en help mei waskjen en oanklaaien.

Foar jo frou.

Oh ja, de dagbesteding, ja.
Ja, hè, dus dat is miskien ek wol even, dat is wol op sich leuk om mei jo frou te bepraten. Uh, dêr kin, hè, jo frou kin ek in dei meirinne. Even sjen hoe't it befalt.
Oh ja. Ja, dan is it wat leechdrompeliger.

Frijbliuwender, ja.

Dan kin se even sjen, ja, ja.

Oh ja. Ja. Ja, presys, graach, ja, ja.
Ja. Hoe fielt dat oan?
Ja, dat soe natuerlik al wol, wol de helte skele natuerlik, ja. Ja, dan hast wol it idee datst even wat romte krijst, even wat lucht. Ja, ja, bin benijd oft it wat, hoe't it yn 'e praktyk sil natuerlik. Want ja, we ha sa no en dan ek wol wat help fan de bern natuerlik, dus hast wol it idee dat der wol minsken om dy tinke, ek wol de buorlju natuerlik dy't ús helpe.

Mei de boadskippen bijvoorbeeld. Ja, it is, dat it sa struktureel, hast, it klinkt, dat se deis opropber binne, no, dat is wol even in feroaring liket my. Ja, ik wol it hast net, it wol my hast net oan.
Nee, nee. Nee, dat snap ik, nee. It kin trouwens wol wêze dat, hè, dat jo bern, dat dy wol belutsen wurde by de wykferpleechkundige of by de thússoarchorganisaasje as in kontaktpersoan dus.
As in kontaktpersoan, ja.

No, goed, dat moat dan ek mar, ja.
Ja, dan mei it ek, hè. Uh, mar hawwe jo fierder noch fragen of soargen of dingen wêr't jo mei sitte?
Ja, dat. Hast foar my yts fan in papierke, dat ik even wit wat ik mei de bern beprate moat? Want dat rint my eigentlik helemaal oer.
Ja, no, dat snap ik. No, ik tink dat jo it bêste even earst beprate kinne, dat soe wol moai, in hiele moaie ynstek wêze kinne, dat jo sizze dat jo hjoed dit petear hân hawwe mei my.

Omdat it gewoan minder goed giet mei jo frou.

Dat, dat sil ik dwaan dan, ja.
Dan soe ik earst gewoan rêstich jo ferhaal dwaan fan no ja, ik merk dat mem steeds minder goed rinne kin. Mem hat steeds mear lêst en ik moat steeds mear dingen oppakke en it slagget my net mear. En dan meie jo wol hiel earlik wêze fan it slagget my gewoan net mear. Jo nimme de bern niks kwalijk, mar it slagget jo gewoan net mear.
Nee, nee, presys. Dat is gewoan wat der is natuerlik, ja.
En dan kinne jo gewoan beprate wat we hjir ek besprutsen hawwe. Dus hè, dat der thússoarch regele wurdt. Hè, dat de bern dêr ek wol gewoan by belutsen wêze meie. Uh, dat, dat, no ja, dat soe ik trouwens wol earst ek mei jo frou, hè, dagbesteding, soe ik earst even mei jo frou beprate.

Want uh, en jo hoege dan fierder net te sizzen tsjin jo bern, jim moatte mear dwaan. Mar ja, de bern fiele dat dan sels ek wol oan fan oh, we moatte even in stapke by sette, we moatte even faker even mei heit belje, hoe't it is, ja.
Ja, presys, ja. Oké. Nee, dan wit ik dat ek even.
Ja, mar jo hoege, jo hoege jo fierders net skuldich te fielen ofsa.

Even op 'e kofje, en dan seit se, hoechst dy net slim of skuldich te fielen. It giet sa't it giet en ja, dat heart by de leeftiid natuerlik. Ja, dat sis ik ek wol altyd fan ja, dat heart ek wol sa. Mar ik ha leaver gewoan dat it wat flotter rint, dat, miskien, ja. Dat it gewoan slagget.
Ja, ja, dat hear ik faker, ja. Ja, dat hear ik sa faak. Ik wol sels, ja, mar op in, ja, mar jim binne beide gjin tweintich mear, dus dy tiid fan sels en fluch is wol wat klear tink ik.
Ja, ja, dêr moatst dan oan leauwe, ja. Moatst der ek, moatst deroan, ja.
Ja, ja, kloppet. Ja, dat is ek wol even in proses. Dat hat even tiid nedich, mar ik tink wol dat je jesels no tekoart sjitte soene en je frou tekoart sjitte soene, as jo sizze, ik hâld thússoarch ôf en ik wol dat net en ik sil it sels probearje.
Nee, foar myn frou is dat wol better, ja. Ja, nee, dat is ek wol sa. Dat moat ik echt goed foar eagen hâlde, ja.
Mar ik soe, foardat jo mei jo bern prate, moatte jo earst even mei jo frou prate.
Ja, ja, helder. Helder, ja, hiel helder alles, ja.
Ha jo fierders noch fragen?
Nee, nee, dan, nee, hjir moat ik it ek by litte, want oars dan wurdt it tefolle.

Ja, earst it gesprek mei myn frou en dêrnei even mei de bern en dan.

Ik regelje it fierder, ik wachtsje op jo grien ljocht. Dus jo moatte mar earst even rêstich beprate mei de frou en de bern. En dan.

Op wurkdagen toch, wie de praktyk?

Oh ja, fiif, oké. Ja, nee, oké, dan wit ik it even. Ja, ja, presys.
En thússoarch kin frij flot opstart wurde, dus it is ek net sa, as jo hè, moarn belje, dat it pas oer trije wiken opstart wurde kin.

It is allegear frij flot, dat dat opset wurde kin.

Mar ik wachtsje op jo grien ljocht, jo hawwe myn nûmer.
Ja, dan sil ik even, ja, even myn frou
Ja, dy moat it foaral, dêr moat it ljocht even weikomme, tink ik, ja.

No, dan winskje ik jo in hiel soad sukses.

En dan hear ik wol fan jo.
Ja, is goed. Ja, bedankt. No, sukses hjir noch.
Dankjewol.